Ik ha de lêste tiid in protte, ja, lêst fan myn knibbel en ik ha wat muoite mei it rinnen, ik rin in bytsje wankel en in bytsje, no, wat skeef. Mar dat komt omdat ik op 'e iene foet mear druk gean setten omdat ik merk dat it in soad pine docht foar myn knibbel.
Oké. Dus do hast lêst fan dyn knibbel. En sinds wannear hast dêr lêst fan?
Uh, no ja, ik ha dêr, no ja, krekt wol wat mear lêst fan, mar.
Ha we it dan oer in wike of oer moannen of?
Ja, ik tink hast miskien in healjier?

Mar ja, noch net.
Wat makket datst dan no komst?
No, ik koe it elk jier wol ferdrage, ik tink no ja, ik stel my ek wol wat oan wierskynlik, ik moat gewoan even wer wenne, op 'e bank, even rêstich oan. Mar ik kin natuerlik net stilsitte, dus dan gean je gewoan troch en dan, ik tink no, dit wol toch net de goede kant op gean. Ik tocht we sjogge it even oan, mar.
De pine nimt ta.

En is de knibbel ek dik?
No, ja, ik ha wol it idee, as ik myn knibbels neist elkoar sjoch, dat hy wol dikker is, want it is myn linkerknibbel en no, ik bin ek linkshandich, dus normaal is myn linkerfoet wat tinner, mar no merk ik wol dat dy oan 'e dikkere kant is.
Ja, is hy ek waarm?

Nee, net dat ik wit, ik ha der gjin, dat ik tink fan oh, dêrom kin ik safolle pine derfan hawwe. It wie gewoan yn ien kear, it woe gewoan hiel presys fan oh, ik stean net helemaal lekker of dy stap giet net goed. Mar asofst dy ferstapt hiest ofsa.
Nee. Bist fierder net fallen of der wat tsjinoan krigen of?
Net dat ik my kin heuge.
Oké. En wêrmei wurdt it slimmer, de pine?
Uh, no, as ik oan it bewegen bin en dan, no ja, as ik gewoan begjin mei bewegen dan, ja, de earste stappen, tinkst ja, hast der wer lêst fan. En nei de tiid, dan bin ik klear, dan trekt it der ek wer helemaal yn, dy pine. Mar ja, it sjit ek wol in bytsje nei boven ta, rjochting myn skonken. Ja. Dus dat.
En merkst it dan ek yn 'e rêch? Krijst dan ek klachten yn 'e rêch?
Uh, yn myn ûnderrêch, of gewoan? Ja, ja, it is wol, it fielt wol asof dat.

Dat sjit soms wolris wat troch.
Hé en yn 'e nacht, hast dan ek lêst fan dyn knibbel?
Ja, ik lis net mear lekker. Ik kin dan op in gegeven momint, dan lis ik krekt goed, en dan lukt it my wol, mar ik wurd wol in pear kear per nacht wekker omdat ik dan wer net goed lis, en dan moat ik my wer draaie. Ja, dat wol ek allegear wer minder omdat it gewoan pine docht bewege, dan ja, sliepen giet dus net sa goed, nee.
En wat nimst derfoar, foar de pine?
No ja, ik probearje sa min mooglik oan de parasetamol of ibuprofen, want ik wol ek net dêr te ferslave oan reitsje ofsa, dat ik net mear sûnder kin. Dus ik probearje net in soad dêroan, mar as it net wol, dan nim ik meastal in parasetamol en ibuprofen samen.
En helpt it dan?
Dan, dan giet de pine wol fuort.
Dan giet it better.
Ja, dan wurdt it wol better.
Oké. Hé, en wat soest no fan my wolle dan?

In nije knibbel, zo!
Ja, in nije knibbel, want ja, dizze docht it dus net mear. En of miskien eventueel in oplossing kwa medikaasje of podoterapy, fysioterapy, gewoan om te sjen dat ik it uh, no ja, better kin krije.
Ja. En dat de pine hast fuortgiet.
Ja, dat it de pine

Nee, no, spitich dat it dy wjerhâldt, hè, yn dyn dwaan en litten. Uh, no ja, we sille even sjen, dan moatte we earst even ûndersykje natuerlik, hè, fan goh, as ik der even nei sjen mei, even oan fiele mei.

Dizze knibbel. Dus it kin, no ja, moat ik it allegear beneame? Hè, it kin wat slitaazje wêze, mar it kin ek artritis wêze, dat it ontstoken is of uh, wiest net fallen, dus minder kâns op dat it allegear wat, dat der skuorkes yn sitte. Dus no, dat. En we kinne dy even nei de fysio stjoere om wat oefeningen te dwaan, om it wat sterker te krijen deromhinne.

Dus earst mar even sjen oft it Even in ontstekingsremmer om te sjen oft dat wat helpt, no? Seidest al ibuprofen, no ja, ik bin sels mear fan fan de naproxen. Dus ja.
Tafallich.
Ja, dêrom.
Ja, dus even nei de fysio ta, dêr even hearre.
En trije kear deis de naproxen ynnimme.
En dat makket neat, dat ik dat de hiele dei troch nim?
No, twa oant trije kear deis. Even sjen, kwa leeftiid soest der in magebeskermer by ha kinne. Dus dat is miskien wol even goed, sil ik even foar dy foarskriuwe. En uh, sille we dan oer twa wiken wer even kontakt hawwe? Om te sjen oft it in bytsje opknapt?
Uh, ja dat fyn ik in goed idee.
Datst fuort even in ôfspraak makkest.
Dan sil ik aanst even nei de baly ta en dan sjoch ik jo oer twa wiken wer.
No, hartstikke fijn.